No, gean jim gong.

Ja goeiemoarn, ik hie even in fraachje. Ik ha nochal lêst fan in dreech en wurch gefoel yn myn fuotten. En, no ik ha der ek al in tiidsje lêst fan. En ik tocht fan no, ik moat toch mar ris even hearre wat it allegear.
Wêze kin.

Ja, eigentlik wol de, no de hiele foet. Ik ha der foaral oan it ein fan de dei in soad lêst fan, as ik dan as ik wat rûn ha, of stean. En nachts kin it dan ek wol echt fan dy krampen of.
Fan dy vermoeide benen ja.
Ja, dat ik se even bewege moat, en dan, ja, is it wer better, ja, ja.

No ik ha in kantoarbaan, dus ik sit wol in soad. En ja, dus ik beweech it ek net, net sa't it wêze moat, mar. No ja dat falt wat tsjin.
En fielst dat foaral yn dyn kûten? Of sit it ek heger yn dyn bovenbeen?
Ja beide eigentlik wol.
Dêr hast ek wolris lêst.
Ja, ek wolris. Ja it kin ek troch myn hiele foet wol striele, ja ôfstriele. En ik ha ek wol, hè, dat wurdt ek steeds slimmer, dat sjogge je ek wol, fan dy spatieren op myn fuotten.

En ik sjoch ek wol dat dat uh, no dat se grutter wurde en dat ik der mear krij en no ja ik wit net oft dat.

Uh, no ik wit tafallich dat myn omke dat ek hat en myn heit. Dus dat it wol wat yn 'e famylje sit. Mar ja.
En it kût op sels? Is dat ek hiel dik? Of waarm? Of read?
Wol read. It kin wol read wurde ja.

Wat skilferich, en ja. ja.
Bist net benaud.

Nee. Okee.
Nee op sich net, nee.

Nee dat leau ik net, nee, nee, nee.
Nee, okee. Dus dat kinne we wol fuortstreekje. Ja wist, wy binne no simmer, en yn 'e simmer dan dogge we eigentlik net hiel folle oan spatieren. Want asto nei it sikehûs giest, dan hè, dogge se dêr in behanneling foar en dan moatst hielendal ynswachteld wurde. En as it dan sa waarm is, dan wurdt der hielendal niks dien oan spatieren. Want it hinget op sich niks, it is lestich en ferfelend, mar yn 'e simmer operearje se gjin spatieren. Dat dogge se eigentlik wer fanôf de hjerst.
Okee. Mar ik kin, wurdt it ek slimmer, spatieren, is it sa, want ik ha no wol it idee dat de ôfrûne tiid wol dat ik mear krij, mar dat giet ek allinne mar troch sis mar of?
Ja, ja dat snap ik. Watst wol dwaan kinst, hè, en bewege is sowieso goed, en ik wit net oftst wolris heard hast fan dy soart steunkousen, ja it klinkt natuerlik do bist noch jong, dus hast se leaver net oan, mar hè, ast in kantoarbaan hast en hast in lange broek oan sis mar, dan kinst der hiele moaie elastyske kousen foar krije. Kinst bijvoorbeeld nei de HEMA gean, dêr hawwe se fan dy spesjale vliegtuigkousjes neame se dat. Kinst ek, wit net oftst dat kenst, STOX. Dat is ek in hiel goed, dy jouwe echt kompresje, hè om dy druk ek wat terug te drukken. Dan hast der minder lêst fan namelijk. Foaral omdatsto in protte sitst.
Okee, want dy druk soarget dan foar myn klachten.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

En dat is de iennige mooglikheid sis mar by dizze klachten om it echt te ferhelpe is in operaasje?
Ja, mear bewege, ja foar no mear bewege en eventueel hè fan dy steunkousen drage.

Ja der binne ferskillende mooglikheden hè. Sy strippe se leau ik wolris, dan lûke se it derút, mar ja dat is ek net myn.
Nee, sa. Dus dêr moatte je dan.
Dus, der binne ferskillende dingen, of se spuitsje se, dogge se ek wol, dan spuitsje se der floeistof yn. Dus dat hinget der fanôf hoe fier it is, hoe't it derútsjocht, no ja dat moat de vaatchirurg natuerlik dan beslute.
Ja. En as ik no tot dy tiid, want ik ha der, hè, foaral nachts bêst wol in soad lêst fan, dat ik echt wol wekker lis, wat, ja, binne der noch, sa kinst ris in paracetamol nimme, of ris wat oars, of.
Ja, ja op sich mei dat wol. Ik tink net, foar de spatieren sels sil it net helpe. Hè, it is mear foar dyn klacht, de pine. Hè, datst dêr lêst fan hast. Dêr sil dat, hè, dat sil ûnderdrukke. Mar dy kousen moatst ek net nachts dragen gean, der nimst allinnich oerdeis dochst se oan.

Ik tink ast dat oerdeis al dochst, datst nachts ek folle minder lêst derfan hast.

Dus dat sil seker helpe.
Oh, dan moat ik dy sowieso mar.
Hè en ast dan seist fan ja ik wol no in ôfspraak, of wy planne dy no yn, of do seist ik kom of ik belje bijvoorbeeld oer in pear maand even wer werom as de simmer west is. Hè en dan, datst dan even langskomst.

Hè, dat mei ek.
Ja, nee, graach. Dat is tink ik wol handich dan, om dêr ris nei.

Want dan kinst dêrhinne belje en dan kinst dy ôfspraak ek fêst meitsje. Dat is miskien ek wol sa handich.
En dat kin gewoan yn de buert wol?

Dus dêr bist frij yn. Hinget in bytsje fan ôf wêr'tst wennest.
Ja, nee dat is maklik.
Ja. No ik ha nije wike tongersdeitemoarn noch wol in plakje.

Ja? Ketier oer tsienen?

No, wat is dyn geboartedatum?
Ien januari njoggentjinnjoggentich.
Ja. De Vries, kloppet dat?

No, dan sjogge we dy dan. De tongersdeis, moarn om ketier oer tsienen.

Ja? No, tot dan.